Goeiemoarn, mei de assistinte fan de húsartsepraktyk.
Ja, jo prate mei Jan de Boer fan Koudum. Ik belje even omdat ik in soad lêst ha fan 'e fuotten.

Uh, der sit in soad pine yn, in soad wurgens en uh, ja, ik ha der al in skoftke lêst fan. De pine is it slimste, ja, nei in lang skoft stean of as ik in hiel ein rûn ha. Uh, en de fuotten rôlje no eins in lyts bytsje wat nei binnen ta. Se stean wat platter as eartiids, dus dy holte dy't yn 'e midden fan 'e, fan 'e fuotten stie, dy is wat fuort liket it wol. Uh, en dêrtroch ha ik wat, ja, fyn ik it dreech om myn lykwicht wat te finen. Ik bin gau út balâns en ja, ik merk, it beynfloedet myn rinnen en myn funksjonearjen en ja, myn rinpatroan feroaret en dat fyn ik dochs wol hiel ferfelend. Dus ik tocht, ik belje mar even.

Bin ik toen oan operearre en uh, eins is it noait hielendal goed hersteld.
Nee, mar do joust wol oan dat it no yn beide fuotten sit.
Ja, it sit yn beide fuotten.

Mar ik ha allinnich de rjochterfoet toen brutsen.
Ja, dus hè, dat stiet dêr dan wol bûten fan.

Hè, dus dêr kinst wol in streek troch sette sis mar, dat hat dêr neat mei út te stean. Mar uh, goed datst bellest en ferfelend datst dy klacht hast. It klinkt in bytsje datst wat lêst hast fan uh, trochsakke fuotten sis mar, hè.

Nee, in soad op skuon gewoan en ik draach ek kuierskuon mei spesjale soalen.

Oké, dus dy hast ek al.
Ja, dy ha ik al.

Mar eins hellet it noch net in hiel soad út. En ik rin in hiele soad want ik wurkje yn 'e hoareka as ober.

Ja, ja, dat begryp ik, ja. En wat hast mei dy podolooch ôfpraat? Want hoe lang hast dizze soaltsjes no?
Ja, ik tink yntusken toch al trijenheale moanne wol.

Dan hiest dêr wol no, hè, ferbettering op fiele moatten.
Dat hie ik wol ferwachte.
Dus eigentlik hè, is it ek ferstannich datst even mei him of har bellest, fan goh, ik ha toen dy soaltsjes krigen, mar ik fiel noch eigentlik gjin ferbettering. Dat is wol fan belang dat hy of sy ek wit, hè.

Faaks is der mear oan 'e hân, sei se.

Dat liket my dan hiel ferstannich.Uh, hast in bepaalde tiid datst seist, dat fyn ik dan wol handich?
Makket my net in hiel soad út, want ik.
Nee, do kinst wol oanpasse.
Ik bin op it heden thús fan it wurk omdat de pine dochs wol hiel slim is.
Dat is behoarlik wat dan.

Dus it soe moai wêze as ik sa gau mooglik delkomme kin.
Ja, dat begryp ik.
Mar ik begryp ek dat dokter it drok hat.
Ja, en nimst no wat foar de pine?
Ja, ik nim parasetamol. Dat ha ik, no ja, fjouwer kear deis doch ik dat. En dan twa, twa piltsjes per kear.
Ja, no, dat dochst al hiel goed.

It nimt allinnich de skerpe rantsjes der wat ôf, ja.
It is net dat it echt wûnders docht ofsa.
Nee, no, dan is it sowieso ferstannich datst even komst, want hè, ast noch steeds pine hast troch dat hinne, fan de parasetamol, no, dat is net sa't it heart.

Uh, ja.
Mar tinke jo dat it normaal is, dat ik sokke klachten ha nei in brutsen foet? Of, jo sizze it stiet der hielendal los fan, it heart der net mei te meitsjen te hawwen.

En uh, dan binne wy de earste stap.

En hoe, hoe ûntstean dy? Wat hat dêrmei te meitsjen? Witte jo dat?
Ja, hoe ûntstean platfuotten? De iene hat der ek wat sneller lêst fan dan de oare, goeie fraach. Ja, wat is dyn leeftiid? Hoe âld bist?
Ik bin fivenfjirtich.
Ja, no, dat is op sich noch net hiel âld. Hast ek lêst fan dyn dikke tean, dat dêr ek sa'n dikke knobbel sit? Of falt dat mei?
Ja, hy stiet wat nei binnen ta en der sit in dikke knobbel by ek, ja.
Ja, dat heart ek allegear wat by doorgezakte voeten. Dus dat is wol ek in reden.
En komt dat dan omdat ik te folle rûn ha of júst net beweech, net genôch beweech?

Ja, mar ik ha wol oergewicht.
Oh, ja.

Ja, je witte it hè, yn 'e hoareka.

Unregelmjittige tiden en jo ite gauris even wat op 'e saak en dat is faak net al te sûn.
Nee, nee, dat begryp ik. Ja. Oh ja, goed datst dêr sels al in bytsje oer neitocht hast. Uh, dat kin miskien wol in reden ha. Hè, dat hat niks mei datst in protte rinst út te stean. Op sich moat dat gewoan goed wêze.

Hè, je ha ek noch berntsjes.

Dy binne noch jong en dy ha it ek al. Dus ja, dat hat niks, nee.
Dus eins ha ik ek in bytsje pech. Sis mar.
Ja, sa kinst it wol in bytsje besjen, ja.

En uh, wat kin ik yn 'e tuskentiid dwaan?
No ja, hast al in hiele protte dien en do nimst al pynstilling en ja, sels seist, myn gewicht is ek wol, dus miskien kinst dêr ek noch in bytsje nei sjen. Hè, datst it ytpatroan in bytsje feroarje kinst. Dat soe natuerlik ek fijn wêze ûndertusken. En dan moatst toch mar even langskomme en even mei dokter oerlizze fan oft dy noch ien of oare opsje hat. Hè, of datst toch noch wer nei in ortopeed moatst of, hè, dat dy nochris even meisjocht. Want dy ha faak noch wer hiele oare ynsjoggen dan in podolooch.

Ja, dat mei, asto seist, dy parasetamol is onvoldoende, mar ja, dan sitst ek wer mei dyn mage, hè, dat wol dan ek wol wer klachten jaan, dus kom earst mar even langs en dan fanút dêr mar even sjen oft it noch nedich is om in oare pynstilling te jaan.
En wannear ha jo, hat dokter tiid foar my?
No, moarn wurdt it net, want dan hat er uh, frij sjoch ik, dan wurket er net. En de oare dokter, ja, dat wurdt wat krap. It is ek gjin spoed fansels. Ik begryp dat it lêstich is, lukt it oaremoarn ek?
Ja, oaremoarn slagget wol.
Ja? Dus dan binne we freed. En freedtemoarn om uh, no, kertier oer achten? Kinst wol betiid?

Hielendal goed, oant, oant freed.
Ja, dogge we. Doeg.